Ja, goeiemiddei.

No ja, ik bin hjir, want ja, ik tink dat ik lêst ha fan ischias, ik ha it nedige al op ynternet opsocht en no ja, sa'n pine dy't helemaal yn 'e foet sa útstrielt.

Ik kin eigentlik net iens de iene foet foar de oare krije, sa sear docht dat.

Ja, dat is, rinne giet absolút net, rinne is ûnmooglik, sa pynlik is dat. Sitte gelokkich wol, dan bedarret it wat.

Dan is de pine wat minder en dan is dat wol te dragen. Dus sitte slagget wol, sliepe en lizze ek wol, en dêr bin ik ek hiel bliid om, want nachts, as je net sliepe kinne fan 'e pine, dat soe hiel slim wêze.
Nee, dat is hiel ferfelend as ien sa bot lêst hat. Sinds wannear is dit no sa?
Uh, ja, twa dagen lyn, ynienen begûn it. En no ja, ik soe op ekskurzje, mar ik tink ja, ho ris even, ik moat mei dy ekskurzje moat ik wol rinne. Dus ik wit net oft dit wol kin. Dus ik hie noch in âld stôk fan, fan myn mem en ik tink no, witst wat, dan gean ik even in eintsje de strjitte del om te probearjen oft ik wol rinne kin.

Oft dat ik mei dy stokken rêde kin. Mar dat wie sa pynlik, dat ik koe mar kwalijk thúskomme, sa sear die dat.

Ja, dat rinnen is sear, sear pynlik.
En ha jo ek lêst ûnder yn 'e rêch?
Uh, ja, ek lêst ûnder yn 'e rêch, ja. Mar it is foaral dat it dus sa mâl giet, as it útstrielt yn 'e foet, yn of ja, de skonk yn eigentlik, hè, fan as je rinnen gean.
Ja. Ha ik even in oantal fragen dy't foar myn beleving binne om te witten, uh, dus pinerêch en dat strielt út nei de foet ta. Bin je ek mislik fan 'e pine?
Nee, ik bin net mislik fan 'e pine, nee. It is echt dy pine, foaral dy pinefoet, dy't aldermâlst, ja, dy is alderheislikst. Dat is echt mear as mâl.

Ja, dat is gjin inkeld probleem.
Kin namelijk wêze dat der yts yn 'e rêch blokkearret, wêrtroch je net goed pisje kinne. Dus in hiel protte tinke, watfoar fraach stelt dy assistinte my no wer? Sit in reden by.

Dat fyn ik altyd wol even fijn om út te lizzen. En tot hoe fier strielt de pine troch?
Ja, tot yn it kût eigentlik.
Tot yn it kût.
Ja, tot yn it kût, ja.
En hiene je sels ek al yts naam kwa pynstilling?

Nee, dêr ha ik totaal gjin lêst fan, nee. En ik kin ek gewoan sitte en dat is al sa apart, ik kin ek fytse. Dus wat sitte op 'e fyts en ik beweech, dan ha ik der gjin lêst fan, mar sadree't ik rin.

Dan lûkt it der binnen de koartste kearen mâl yn, ja.
Uh, op sich ha ik no wol in reedlik byld. It is foar my noch wol belangryk eventsjes, ha je ek koarts?
Nee, ik ha gjin koarts, nee.
Nee, want soms kin in akute ontsteking namelijk dêr wat optrede, dus fandêr dy fraach. Wat is no jo fraach oan my op dit momint?
No ja, eins, no ja goed, pine dat is te bestriden mei dy parasetamol, mar ja, kinne je it sa in bytsje, ja, je wurk dwaan mar dan sittend? Want ja, ik woe eigentlik wol gewoan wer troch, ik wol net thús bliuwe.

Nee, nee, nee. No ja, oerdeis kin ik gewoan lesjaan. Dus dat kin ik sittend dwaan.

Ik kin wol in kruk foar de klasse delsette om myn lessen te jaan.

Hoefolle tiid stiet der eigentlik foar, foar soks? Is dat, is dat bekend?
No, it kin bêst wol even oanhâlde. Eksakt doar ik it jo net te fertellen. Uh, no ja, parasetamol nimme tsjin de pine, eventueel kinne je voltaren gel kinne je smarre. Dêr sit uh, diclofenac of ibuprofen yn, dan bin ik even, twivelje ik even welke fan de beide it is, en it werkt fan bûten ôf. Dus dat is mear in bytsje in pleatslike pynstilling. Ja, stel, dat helpt net goed genôch, kinne we ek altyd mei de húsarts oerlizze oft je miskien wat sterkers krije kinne. Waarmte tapasse is altyd goed. Ja, en nei de fysio ta.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
Ja, dy kin helpe mei bepaalde oefeningen troch de pine der wat út te krijen en dan de spieren wat sterker te krijen deromhinne. Dat is natuerlik belangryk, want dy moatte dit eigentlik in bytsje opfange. Ja, en dan is it in kwestje fan tiid.
Ja. En dat is dus echt net te sizzen fan hoe lang oft dêrfoar stiet.
Nee, doar ik jo sa net te sizzen. Ik hoopje yn jo gefal natuerlik net al te lang.

It is natuerlik ferfelend dat je hjir sa'n lêst fan ha.

Uh, stel, je wurde der wol mislik by, dat is in reden om oan 'e belle te lûken. Of dat je derby begjinne te oerjaan, as it pisjen net mear lukt. Uh, wat ik jo noch frege ha. Ha jo ek in dôf gefoel yn 'e bovenbenen? In rijbroekgefoel?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

Prima. Wit ik, ja. Mar it is dus net te sizzen fan no ja, trije wike, fiif wike, seis wike, dat.

Dat is, no ja, net sa moai om te hearren.

Nee, nee.
Ja, in kwestje toch fan tiid.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
Hoe ferfelend ek.

Ja. Ha jo fierder earst ek fragen oan my?

Uh, maksimaal acht riede we oan. Fjouwer kear deis twa, ferdiele je moai oer de dei hinne. Uh, fanwegen de pine, oars komme je steeds ûnder in bepaalde pinegrins komme je dan.

Dus net maanden, want dan is in bywurking fan parasetamol, is dat je pineholle derfan krije kinne.
Oh nee, nee. Dat moatte we net ha, nee, nee.
Dy bywurking hear ik net hiel faak, mar it is in bywurking fan parasetamol.
Oké. No ja, tankewol. Ik sil it dermei dwaan moatte. Ja.

Oant sjen, tankewol.